No, goeiemiddei.
Goeiemiddei.
Fertel, wat is der oan 'e hân?
No, ik ha de lêste tiid lêst fan stiifheid yn myn heup, dan kin it, meastal in bytsje foar hjir, hjir by de lies ûngefear. En uh, no, ik ha der bêst wol in soad lêst fan en dat is foaral hjir by myn rjochterkant en no, ik, it docht gewoan wol wat pine en it is gewoan wat ferfelend mei it daagliks leven, dus ik tocht, ik hear even by de dokter.

No ja, it is wol al in tiidsje dat ik der lêst fan ha, ik tink, no, hast al in jier. Mar it wie earst net sa erch en dan tinkst oh, ferfelend, mar hoe langer ik dermei rûn, hoe mear, mear lêst ik derfan krige.
Dus it is eins al in jier oan 'e gong.

It wurdt eigentlik steeds in bytsje slimmer.
Ja, ik ha wol it idee dat it slimmer wurdt.

No ja, as ik in skoftke stil ha sitten of as ik út bêd kom, as ik, dan merk ik hiel erch dat it wol echt hiel erch ja, pine docht en dat it stiif is. Uh, en as ik gean bewegen, sis mar, in bytsje begjin sis mar, as ik goed wol begjinne, dan, dan ha ik ek wol echt lêst.

Wat opstartproblemen. Ja.
En ast, want do sportst ek tink ik?
Ja, ik doch oan fuotbal.

En ast dan in potsje fuotbal dien hast, sporten hast, hast der dan ek lêst fan?
Ja, dan, nei it fuotbaljen, no, oan it begjin ha ik der al lêst fan en dan wol it wol wer even, mar as ik dan klear bin en nei dy tiid op 'e bank sit, tink ik oh, docht it toch wol in hiel protte pine, dat ik tink goh, dat hie ik net moatte dwaan.
Nee, hé, en wat nimst dan? Wat dochst dan om dan de pine wat te ferminderjen?
Dan gean ik meastal in bytsje oars sitte, in bytsje yn in skeve hâlding, uh, soms nim ik wol even parasetamol as it echt net wol, mar as ik in bytsje kin sitte, dan ha ik der wat minder lêst fan.
En ast parasetamol nimst, helpt it dan ek?

Ja. En wat is no de fraach oan my?
No, ik soe, no, ik tocht tink ik dat myn heup fersliten is, dat is wat ik tink, en ik woe graach tink ik in keunstheup mar ik wit net sa goed hoe dat allegear yn elkoar sit en oft ik wol echt it nedich ha. Dus dat wol ik graach freegje oan dij.
Oké. Uh, komt it yn 'e famylje foar? Datst seist fan der binne mear mei in heup, dy't lêst ha fan hun heup?
Nee. Net dat ik wit.

Ek net, nee.
Nee, oké. En uh, no ja, dan sil ik dy even ûndersykje moatte, hè, dus om bepaalde dingen even te dwaan. Uh, even sjen hear, want stel, do krijst in nije heup, dat kin, hè, want ik hear no wol bytsje oer út fan it is wat fersliten. Uh, dan binne der mooglikheden foar in nije heup.
Ja. Hoe soe dan de proseduere fan in keunstheup derút sjen? Hoe kin ik ien krije, kin dat samar?
Uh, dan silst trochferwezen wurde nei de sjirurch en dy giet foto's noch ekstra meitsjen, dy giet sjen wat der oan 'e hân is. Uh, no ja, sjoen dyn leeftiid is it wol passend om noch in nije heup te krijen, sa'n heup giet ûngefear tweintich tot tritich jier mei. Mei. en der binne twa techniken, hè, jo kinne hjir oan 'e foarkant, krijst in sneetsje, no, dan wurdt er fan 'e foarkant deryn setten, of it kin noch fia de achterkant. It foardiel fan oan 'e foarkant is datst minder luksaasje hast oan 'e heup, hè, dus soest moarns net mear bukke, dan sjit er der net sa gau út. Uh, uh, ja, kinst úteinlik kinst wol gewoan wer fytse, rinne, no ja, in bytsje drave. Leaver net te bot drave, dat is net sa goed foar de keunstheup. Mar skye kinst dwaan, kinst eins kinst dan aanst alles wer dwaan.

No ja, der kinne úteinlik, hè, it bliuwt in operaasje, dus der is in risiko op dat der in ynfeksje of yts dergelijks frijkomt, dus hè, dat infeksje ek op 'e heupproteze slacht, dus dat is sowieso in neidiel. En hy giet net hielendal levenslang mei, hè, dus nei tweintich, tritich jier kin it bêst wêze datst wer in nijenien ha moatst.
Dan moat it wol opnij, it kin net bliuwe sitten?
No ja, it is ôfhinklik fan dyn levensstyl en hè, hoe âld oftst dan bist, hoe folle lêst hast der dan wer fan. Dan kinne je sjen fan goh, wat der noch, en is it mooglik om noch in twadde kear in heup.
Dus echt oan de omstannichheden sjen oft it noch in kear kin.

Mar it kin dat it tweintich tot tritich jier, mar kin it net minimaal tweintich jier?

Mar hoe lang duorret dan, dan bin ik aanst, no, dan ha ik dy operaasje hân en dan?
moatst wol rekkenje op sa'n acht wiken herstel, hè, moatst rêstichoan wer opbouwe mei it bewegen en hè, der moat uh, ynkapselje sis mar, dus it moat rêstichoan opbouwe. Hè, dat dogge we ek mei behulp fan de fysioterapy dy't jo dêryn helpt en ûndersteunt. En uh, dus dat, dat sowieso. En dan yn 'e tuskentiid kinne jo bijvoorbeeld naproxen nimme om de pine wat te stillen, want dat is ek soms wat ûntstekkingsremmend en dat wurket hiel goed om pine by gewrichten.
En no ja, dan ha oerdei tink ik, mar omdat ik letter wat lêst ha, ek jûns, kin ik eigentlik net altyd goed sliepe, mar soe ik dêr wol slieppillen foar meie ha? Of?

No ja, parasetamol.
Allinnich parasetamol.
Ibuprofen soms ek wol.
Oké. Hè, we kinne probearje om te sjen oft we de pine fuortkrije kinne troch dêrmei in spegel op te bouwen, in pear kear deis de parasetamol en de naproxen, hè, en dan nim ik oan dat it sliepen ek al wat better giet. Je kinne soms mei in kessentsje wurkje yn 'e nacht, dus slieppillen is, dat kin, mar it is faak mar koart dat jo dêr ferlet fan ha, profyt fan ha, en op in gegeven momint helpt dat namelijk net mear, nei twa wiken is it lichem dêroan wend, dus hat net myn foarkar.
Nee, oké. Dus dat wurdt net oanrieden?
Soe ik net fuort dwaan, nee. We kinne better earst mei de pynstillers.
Oké, dus dat is foar de pine. Mar ik wol eigentlik it sliten ek wol wat tsjingean, want soe dat kinne komme, dy slitaazje? Want ik wol dan myn linkerheup noch safolle mooglik kinne behâlde.
Ja, it kin in stikje erflikheid wêze, hè, dat kin ik sa no net sjen. Hè, dus jo moatte sowieso foar in foto om te sjen fan hoe is it mei de oare kant fan de heup? Uh, dus ja, ik tink dat we dat earst even ôfwachtsje moatte.
En as it net erflik is, hoe kin it dan komme? Troch in soad beweging of is it gewoan allinnich mar?
No, dêr ha ik net in hiel dúdlik antwurd op.
Nee, oké. Uh, even sjen. En no, acht wiken herstelperioade, mar kin ik nei dy acht wiken dan normaal fytse en rinne? Of?
Hè, sadra je sûnder krukken, beide krukken rinne kinne en jo wer wat normaal rinne kinne, dan kinne jo ek wer op 'e fyts, want jo wolle ek net te gau op 'e fyts, want jo moatte dermei, hè, je moatte wol tidich ôfstappe kinne. Hè, stel, der dyk, dan moatte jo wol tidich stopje kinne.
Ja, want mei dat uh, no, opbouproses wer nei it normale leven, moat ik dan ek oefeningen dwaan of bin ik dan gewoan lekker gewoan chill? Hoe kin ik dat foar my sjen?
Ja, dat moatte jo wol in bytsje opbouwe, dat sil de fysioterapeut dan ek wer mei je ûndersteune, om dat op in rêstige manier wer op te bouwen. Mar it giet yn prinsipe frij snel, ek omdat jo noch bêst wol jong binne, giet it hartstikke, giet it eins noch bêst wol snel, it herstel.

Tink ik, ja.